Goeiemiddei. Jo ha, ik hie lêzen, jo ha lêst fan de rjochterhak.
Ja, ik, ik bin in hurddraver. Mar ja, dat fyn ik hiel fijn en ik, no, ik ha yn ien kear in bulte op myn hak en ik wit net hoe't ik dat foar elkoar ha krigen. En ik tink no, dat giet wol aardich oer en doe bin ik wer draven gien, en no docht it verdorie wer sa sear.
Hoe lang ha jo hjir no al lêst fan?
No, ik tink dat it no sa'n twa wike is. En ik ha it wat rêst jûn, ik tink no, dan mar even net drave. Hè, want ja, bewege is toch better dan stilsitte, mar it momint dat ik wer de skuon oandie en alles, ik tink, dit is net bêst. Wat soe it wêze kinne?
Is it ek, jo seinen krekt tsjin my, it moat rêst ha. Is it ek ferbettere neidat de rêst derby kaam is? Of is it itselde bleaun, of is it slimmer wurden?
It is slimmer wurden, op it momint dat ik myn hurddraafskuon wer oandie, is it eigentlik wer slimmer wurden. Dus ik set myn foet del, ik set der gewicht op en ik knal en it knapt my der sa yn dat ik tink no, dy skuon dy kin ik wol fuortsmite.

No, ik tocht it is in fochtbulkje en miskien in blier ofsa, dus ik hie der al in nulle yn stutsen om it focht derút te heljen mar it, nee, der kaam gjin focht út. Dus yn dat opsicht, it is wol sacht, mar it is ek net sacht sacht.
Nee, en it is ek net, it is ek gjin yltplak wurden?

troch de skoech?
Nee, ek net. Nee, it is hiel nuver.

It is yts waarmer, it is wol, as ik, ja, it is no ja, soms is it dat ek wolris, dan hast fan dy waarmteteannen, fan dy winterteannen? No, sa fielt er in bytsje.
Oké. En even sjen, is dy, wat is de kleur fan de bulte? Is dy gewoan deselde hûdskleur of is dy oars fan kleur?
Ja, no ja, we ha, it is sinne hè, dus it is moai waar en ja, ik rin wol op bleate fuotten, dus hy is ek gewoan eigentlik myn hûdskleur, want ik ha him meinaam yn 'e sinne natuerlik. Dus ik wit net oft it noch in oar kleurke hat. Ja, ik sjoch niks. Miskien sjogge jo wat.

We gean uh, we gean hjir net dwaan, wat it wierskynlik is, is in achillespees, achillessine-ûntstekking.
In achillessine-ûntstekking?
En wat jo al seinen, jo binne fervent hurddraver, hearde ik al. En de oarsaak dêrfan kin wêze, troch wat oerbelêsting, binne jo de ôfrûne pear wiken, binne jo faker gean hurddraven? Langere einen gean hurddraven dan normaal?
Ja, langere einen, want ik ha dy maraton dy't deroan komt. Ja, ik ha dit noch noait hân. Ik bedoel, ik rin safolle maratons en einen om, en ja, dat is toch normaal, fyftjin kilometer op in jûn te draven?
En foardat jo nei de fyftjin kilometer giene draven, wat wie it oantal kilometers dêrfoar? Wie dat uh, wie dat tsien, of wie dat fiif?
Ja, nee, wie tsien. Ja, en as ik dan snel moast, dan wie it fiif, mar as ik mar derút bin.
Oké, en jo dogge wol altyd gewoan in goede opwaarming fan te foarren?

Ja, dat is, dat kin inderdaad. Uh, ja, en dan is natuerlik de fraach, wat kinne wy hjirtsjin dwaan. Uh ja, dit is eigentlik yts wat in bytsje fansels oerdwaan moat en troch rêst. En ja, ik snap dat dat foar jo, ik kin begripe dat dat foar jo hiel dreech is, rêst, wat jo al seinen, jo wolle it hûs út drave en altyd mar, altyd mar hinne en wer te gean. En it is inderdaad wol yn dit gefal, rêst is de grins hjir yn dit gefal.

Uh, dat is ôfhinklik fan uh, hoe, hoe't it genêst. En sjoch, it kin natuerlik wêze dat it oer in pear, dat it mei rêst, dat it wer goed is, mar wat dan wol it gefaar wêze kin, is as jo der dan yn ien kear wer, pats boem yn ien kear trochgean, ast bygelyks de fyftjin pakst, kin der wol foar soargje dat it wer opkomt. Myn advys yn dit gefal is wol, faak is it better fan net. Eventsjes, ik snap dat it hiel min is om te hearen nei de hoeveelheid training dy't jo al dien ha.

Mar it is wol, it is wol, it is wol it bêste om dêr net te folle op te rekkenjen om dat, om dat te gean dwaan.

Yn prinsipe is it net yts dat weromkomt, mar it kin wêze troch oerbelêsting, dat it wol wer weromkomme kin. Mar dat is itselde as mei de gryp, dat krije je, dat kinst ek krije, en dat krijst, it jier derop kinst it ek wer krije. En, mar, it is net yts wêrfoar jo uh, no bang hoege te wêzen, dat jo net mear dingen dwaan kinne. Gewoan kalm oan, langsum opbouwe nei it âlde nivo en dan fanút dêr wer fierder te gean.
Pfoe. En ja, mar ja, sjoch, ik slikje noait medikaasje ofsa en ek gjin pynstillers. Soe dat yn dit gefal foar de sinne helpe? Foar dizze ûntstekking dy't deryn sit?
Pynstillers, parasetamols, dy ha wol, dy wurkje ek ontstekingsremmend, dy hâlde, ontstekingshierd, wurdt dêrtroch wat minder, wêrtroch jo wol wer better rinne kinne, dat wol wat mear gewicht op sette kinne. Mar it is net dat it in wûndermiddel is dat it yn ien kear wer better makket. Mar it soarget der wol foar dat it uh, dat it net ferstiivje kin, dat it gewoan wol, ja, uh, noch wol brûkt wurdt.
Oké. En de skuon, dy kin ik gewoan oandwaan?

Oké, en miskien better op bleate fuotten, of slippers? Of wat soe dan it bêste wêze?

Ja, myn hurddraafskuon no wol, mar ja, dat is ek logysk, want dan gean ik metien te draven. De gewoane skoech, ja, it is mar krekt watfoar waar oft it is. Ha ik de hege skuon oan, ha ik de lege skuon oan, it is sa wikseljend.
Mar by de normale skoech is it dus folle minder, of docht it wol of net sear?

Uh, dy hurddraafskuon dy't jo kocht ha, hoe âld binne dy? Ha jo dy krekt nij? Of?
Nee, dit binne myn âldsjes, dy't ik no oandoch, ja, ik tink dat ik se no trije jier op draaf, op dizzen. Binne noch hartstikke goed.
Oké, it koe wêze dat jo nije skuon kocht hienen uh, dat dy eigentlik gewoan net lekker sitte by de achterkant fan 'e foet wêrtroch't der wat irritaasje ûntstean kin by de pees. Mar ja, op de skuon dy't goed ynrûn binne, hearst dat net by te krijen.
Oké.
En yn dit gefal bin ik bang dat it in bytsje, uh, oerbelêsting is. Dat de pees gewoan wat irritearre rekke is, troch it wat yntinsivere trainingsskema wat jo no ha.

Ik soe inderdaad wol de fiif kilometer, wol bliuwe bewege, dat soarget foar, dan bliuwt it goed trochblieden, en kinne jo, en sil it ek faak wat sneller genêze en probearje wol altyd normaal te bliuwe rinnen, want oars dan, uh, gewoan normale bewegingen te meitsjen, want ast dat net dochst, dan ja, kinst dat oanleare, omdat dat fijn fielt. Om ja, om miskien wat minder op de hak te rinnen yn stee, datst op de bal fan 'e foet giest rinnen. Mar probearje wol de normale beweging oan te hâlden.

Nee, ik bin net sa'n hurddraver. Moat. Fan. nee, uh, even sjen. en uh, ik soe sizze, ja, probearje inderdaad uh, noch wol gewoan te bliuwe bewegen en safolle mooglik it normale oantal hâlde en langsum wer op te bouwen. Bouwen. en ja, it kin wêze dat it noch wol slagget foar oankommende moanne om dy maraton te dwaan, mar ik kin dêr gjin belofte oer meitsje. Meitsje. want it kin ek wêze, dat it yn ien kear wer yn ien kear wer troch, dat it dan wer weromkomme kin. Kin. dus ik soe even, ja, in bytsje ôfwachtsje en even sjen hoe't it giet. en dan oer in wike wer even, wer even oernij sjen oft it better is of net.

As uh, de bulte bliuwt of hy wurdt grutter of hy wurdt echt hiel waarm, dan wol ik graach dat jo wol wer weromkomme. Want dan kin it wêze dat we miskien toch, miskien nei antybioatika sjen moatte yn stee fan allinnich mar de parasetamol, omdat it miskien noch wat in slimmere ûntstekking is. Mar as it net goed fielt, wês net bang om te skiljen, uh, dan kinne we faak miskien ek fia de telefoan wol even wat beprate. Mar as jo it net fertrouwe, dan ha ik wol, ha ik wol graach dat jo gelyk oan 'e bel lûke en dat jo wer delkomme.
No, dan dogge we dat mar. Dan sil ik it poatsje omheech hâlde.

Oké, no. Nee, dêr bin ik ek net in persoan foar. Komt dat goed.
Hartstikke goed. Ha jo noch oare fragen?
Nee, hear dat is it dan. Tankewol.
Goed.